No, goeiemiddei.

Tankewol, ja.
Uh, kinne jo my fertelle wêrom't jo hjir kommen binne?
No ja, ik ha hieltyd lêst fan myn earm. Hè, dy fljocht hieltyd út it potsje. En dat is no al in kear, ja, al fiif kear tink ik? Yn trije jier. No ja, dat is bêst wol wat faak. En sjoch, ik follybalje hiel graach en dat is dan lêstich, as dat dan bart. En dan tink ik ja, ik wol dy hobby eins, hè, it is ek wol goed om te sporten, dus ik wol graach wol sporten bliuwe. Dus no is it in bytsje, ja, wat moatte je no dwaan, hè? Wat, ik ha fansels by de fysioterapeut west en dan giet it wol wer, mar ja, no is it alwer in kear misgien. Dus dêrom ha we ek foto's meitsje litten. Dus ik bin wol benijd hoe't dat derút sjocht. Haw ik wat in ôfwiking oan it skouder? Of is der wat, ja, of brûk ik, follybalje ik ferkeard ofsa? Ja, wat fanatyk? ik wit net wat it is, mar.
Want it gebeurt meastal by it follybaljen?

No ja, dan moat ik earst, ik wit net, dan sette we him wer werom.
Dat dogge jo sels?
No, de lêste kear ha we it sels dien, ja. Mar doe seine se al fan ja, it is no sa faak bard, lit no mar ris even foto's meitsje, want uh, ja, dat woe ik sels ek wol, want ik tink ja, it is natuerlik, sjoch, ik kin him wol weromsette, mar hast der wol lêst fan en dan doar ik earst net te follybaljen fansels.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

No, al in jier as trije.
Ja. En dus fiif kear gebeurd, seine je.
Ja, dat is wol twa kear yn it jier hast, ja.

Dat is wol faak, want de oaren ha dat net.

Dus wol wat nuver.

Uh, ja. No ja, dan tinke je dat it dêrfan kommen is. Hè, dus, ik wit dan net wat der it earst wie. Nee, miskien ha ik wol, ja, sjoch, it oare skouder ha ik net. Mar it is it rjochter, en ik bin ek rjochtshandich, dus ja. Dan witte je net hoe't it mei de linker, as it dêr, as ik links wie, ja. As it dêrmei te krijen hat of net. Ik ha net it idee dat alle, alle gewrichten hiel slop binne ofsa.

In hiel spesifyk punt, ja.

Ja, foar de foto's. En ja, dêr bin ik dan wol benijd nei.

Nee, dat ha ik net dien. Ik tink no ja, lit ik dat mar net dwaan, want dêr wurde je faak ek net gelokkiger fan. Dus uh.

Ik tink, ik jou it oan de deskundigen.

Om te sjen, no, hoe sjocht it derút? Hoe, hoe is jo beweechlikheid fan 'e earm?

Sjoch mar ris wat fierder.

Ik kin hjir ek neat mei. Hè, it knapt dan altyd wol wer in bytsje op, mar it, ja, hè, it saksearret even in bytsje mar dan nei in pear dagen tink ik no, it is noch net hielendal noflik.
Nee, nee. Nee, ik sjoch op de foto in, no ja, eigentlik gjin ôfwikingen.
Oh, dat is wol moai nijs tink ik.
Ja, ja. Mar it, hè, ik hear wol dat it regelmatich gebeurt.

Hè, dus ik tink toch dat dy, de bannen hiel slop wurden binne wêrtroch dat, no ja, der gau út sjit.

Oké. Want ik ha ek wolris heard, dat ien, dy krige dan in spuit en dan prikten se dêr wat yn. Ik wit net krekt wat dat wie, mar miskien is dat mear mei artroaze ofsa hear, dat wit ik net.
Ja, der binne wol oare behannelingen wêr't dat by dien wurdt, mar by dit feit, dat it derút sjit, dan sjit ik mei in spuit eigentlik net safolle op.
Nee, hè? Want dat helpt altyd wol drekst.
Ja, presys, ja.
Miskien by my net.
pynklachten inderdaad.

En dan moat ik even tinke wat we mei dy, mei dy bannen dwaan gean, want ik bin no eigentlik oan it.

Ja, no, betink mar wat.
Ik gean hiel even, hiel even googlejen.
Ja. Ja, hast mei knibbelbannen ek wol fansels. Ik wit net wat se dêrmei dogge, sette se dy fêst of is der toch ek uh, in kwestje fan in soad fysioterapeutyske oefeningen? Of?

No, it is net stikken, dat seachst op 'e foto's ek wol.

Ja, en ik tink dat der ek wol, wol in skuorke yn 'e bannen ûntstien is, wêrtroch't dat noch makliker oprekt, en mei sa'n operaasje kinst dat wer moai oan elkoar fêst sette.
En, en soest dan de bannen in bytsje ynkoartsje ofsa? Krekt as mei, ja miskien kin dat? Dat dy dan ek wer wat strakker sitte ofsa.
Ja. Nee, we moatte echt wer oan elkoar fêst sette, ja.
Ja, wêr't dat skuorke sit, dat moat wer even goed fêst, ja.
Ja, presys, ja. Hè, dat hecht oan elkoar fêst.

Mar ik tink dat dat foar jo wol in hiele moaie opsje wêze soe.
Ja, better as sa wat omsukkelje en dan alle kearen mar wer dy fysioterapy en dan.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

Ja, it is wol hinderlik, want ik bin rjochtshandich en dat is wol de rjochterkant. En hoe sit dat dan mei sa'n operaasje, hè? Dat sil wol net in hiele lange operaasje wêze tink ik?
Nee, de operaasje sels duorret net sa lang. It kin meastal fia in kijkoperaasje, en it is foaral it herstel dat wol lang duorret. Wat ik sei, hè, mei de fysioterapeut sille je oan 'e slach moatte en dan binne je faak wol, no, in healjier fierder foardat je echt helemaal wer.

Op in gegeven momint kinne jo dan alwer sels wol wer wat brûke, hear. Mar foardat je echt wer helemaal goed de earm omheech krije kinne.
Nee, foardat ik wer even smashe kin, sil dat wol even duorje, ja.
Ja, presys, ja. Dus dat is wol even in ûndernimming.

Hè, by it delkommen ensa. Mar dit, ja, net ien fan myn kollega sporters hat dit hân, dus wy wisten it allegear net sa goed wat we hjirmei oan moasten.

We hawwe foar dizze operaasje wol in lange wachtlist.

Dus dan kin ik aanst in jier net follybalje.
Nee, no, dat kinne je wol op rekkenje inderdaad, ja. Dat is wol it advys, om it follybaljen earst even te litten en te wachtsjen tot der in plakje komt.
Ik kin better in tinksport.
Ja, ja. Presys. Coache, even langs de kant stean.
Ja, ja, miskien is dat noch wat, trainer ofsa.

Nee, hè, dus as jo dêr straks mei akkoart gean om op de wachtlist, dan ja, jo soene yn 'e tuskentiid ek mei de fysioterapeut ek oan 'e slach kinne om it wol in bytsje.
Oh ja, dat it alfêst in bytsje steviger wurdt ofsa?
Ja, en dat it wol, wol soepel bliuwt sis mar. Dat is wol ferstannich.
Ja. No, dat is, ja, dat is miskien wol in goed idee, om dat alfêst mar te dwaan, want uh, dan, dan stappe je ek wat steviger de operaasje yn tink ik.
Ja, seker. Dat helpt je echt yn it herstel nei de tiid.

Ja, presys. En dan hoopje ik inderdaad, wat jo sels seinen, dat healjier, dat jo binnen it healjier operearre wurde kinne.
Ja, dat, ik tink wol dat it hjir. Ja, en is dat dan ek in operaasje ûnder narkoaze? Dêr ha ik wol wat in hekel oan, soe dat ek oars kinne?
Ja. De hiele operaasje hoecht net per se ûnder narkoaze. Nee, kinne we pleatslike ferdôving, ja. Hè, en, no ja, it gebeurt fierder wol op itselde plak, hè, op de operaasjekompleksen. En dêr sil der ek even herstel fan nedich hawwe. Hè, want der sit ûngefear fjouwerentweintich oeren, bliuwt dy ferdôving deryn sitten.
Oh ja, dus dan moat ik wol ek in nacht op rekkenje miskien.

Ja, ja. Jo krije earst in sling om, hè, dêr.

Ja, ja, dit is mear sa'n bân.
Sa'n blauwe sling is dat inderdaad.

En dan meie jo earst uh, twa wike helemaal net brûke, dy earm.

Fandêr ek de sling, omdat wat makliker is.
Ja, datst derom tinkst fan net brûke.

No, dêr kin, ja, as der toch in healjier wachtlist is, dan kinst no noch net minsken foar freegje, mar ik sil wol ris even om my hinne sjen wa't ik dan dêrfoar ynskeakelje kin.

Ja, ja.

Dat rêdt him grif wol, ja.

No ja, dan moat ik it ek op it wurk fertelle, want dan kin ik dêr ek even in skoftke net hinne.
Nee. Watfoar wurk dogge jo?

Dus dat is wol even, mar ja, moatte se mar oplosse.

Ik kin it ek net helpe, hear.

Ja, as se bepale wolle mei al dy minsken mei dy hobby's en dat sporten, hè, is der hieltyd wer ien, dy hat wat. Hè, mei de fyts oer de kop en no, dan tinke je follybal, ja. Se binne net sa wiis mei dy sporten wat dat betreft, mar ja, oan 'e oare kant, ja, de bern wollle se ek oan it sporten ha.
Ja, presys. Ek belangryk om de fitaliteit.

Ja, mar goed.
Mar jo helpe josels?
Ja, ja, mei my mei, dus dan moatte je wol in kear.
Ja, seker.
Even wat dwaan, ja. No.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

It is dus hânwurk, ja.
Hè, op oare gebieten wurdt de robot al wat mear ynset, mar dat wurdt hjir noch net echt dien, nee.
Nee, no ja. Dat, it is sa't it is, ja. Fyn ik, ik kom der net ûnderút en it moat mar barre tink ik.

It moat mar wêze. Ja. Ik sjoch der net nei út, moat ik sizze, mar ja. Dit is ek neat.

Dat krije jo foar de earste perioade ek mei.
Oh, dêr hie ik ek net op rekkene. Nee, ik tink, no, in bytsje fysio fan te foarren, yn it foar al fysioterapy en dan dêrnei en dan ja. Och.

Dus ek noch in soad, ja.
Ja. Hè, dêr spylje we wol op yn troch uh, ja, dat binne in soad morfinepiltsjes uh, jouwe we mei. Uh, en dat sille we dan ek noch mei jo besprekke, want dy piltsjes binne ek wol wat ferslaavjend, dus dat is wol belangryk om dêr wiis mei om te gean.

Nee, presys. Hè, mar dêr wurde je wol goed oer ynformearre.

Ja, dat soe moai wêze.
Dat soe it moaiste wêze. Kinne je dat ek in bytsje ynplanne, of is dat der, mar ja.
Nee, dêr ha we helaas gjin ynfloed op, nee.

No, miskien dat de direkteur fan de skoalle noch even.
Hy kin it altyd probearje.
Ja, hy kin it altyd even besykje ja. No ja. No ja, it is, it is net oars.

Dan moat it mar tink ik.

Ja, set my mar op dy wachtlist.
Ja, en as it hast safier is, dan komme der noch in oantal ôfspraken, hè, mei de ortopeed en it ferpleechkundige spreekuur folget dan noch.

Miskien dogge we it ynmiddels dan wol mei in robot.
Ja, wa wit, ja. Ja, dus dan, no ja, dat hear ik dan wol, as it sa fier is.
Ja, ja, seker. We hâlde kontakt en ik hoopje dat it net al te lang duorret.

Nee, ik soe advisearje om it follybaljen echt even te litten, ja.
Dêr wie ik al bang foar. No, dan moat it mar. Ja, goed. No, tankewol.
Ja. Goed.